No, ik ha wol lêst hear.
Ja? En wêr ha jo lêst fan?
Zo. No, ik ha fannacht gjin each tichtdien.

Nee. It wie sa'n pine.

En wêr sit dy pine?
No ja, ik bin mislik en ik kin net draaie en it is blau en ja, ik fyn der helemaal niks oan.
Nee. Nee, kin ik my foarstelle. It is ek gewoan noch mar krekt lyn.
Ja, no ja, ik seach ek wol wat tsjin de operaasje op mei dy narkoaze ensa.

Ja, ja. Operaasje is yn ieder gefal goed slagge. Ja.

Seit niks oer jo klachten, mar de operaasje is goed slagge. Dus it is ferrûn sa't de dokter it graach ha woe, no, dat hat hy jo ek ferteld, hè, doe't je bykamen.

We kinne straks noch wol even sjen oft we de arts even freegje kinne oft de sealarts even freegje kinne oft jo wat primperan krije kinne foar de, tsjin de mislikheid, want dat is natuerlik net lekker.
Ja, want as ik spuie moat ek, ja, it docht drekst sa sear, want ja, je hiele lichem beweecht natuerlik mei en no ja, ik lis hjir ek op seal mei allegear minsken. No, dêr fyn ik ek helemaal niks oan.

Ja, ik fyn it, ik wol sa gau mooglik wer nei hûs as it kin.
Ja, ja, en witte jo wat, ek hoe't it trajekt der útsjocht? Om wer nei hûs te gean?
No, se ha it wol ferteld, mar ik wit it eigentlik net mear.
Nee, want eins is it tsjintwurdich sa dat it eins, no, binnen, no twa, trije, dagen eins, rinne kinne.
Oh, en no is it de twadde dei, mei ik dan no wer nei hûs?
No, jo moatte earst sjen oft jo it hjir wat belêste kinne. En uh, dus hoe't it rinnen giet, dus dêr komt de fysioterapeut hjoed ek foar del, om te sjen oft Mar jo meie straks wol út bêd om te sjen fan no, hoe giet dat.

Bêst. Ja, hè, want treprinne dat sil de fysioterapeut ek noch wol mei jo oefenje.
Oh, dat sjoch ik net sitten.
Nee, mar dat sil de earste, dat sil ik ek noch wol it dreechste wêze. En it oanlûken fan de, fan de sokken en fan de hoazzen, dat sil lêstich wêze. Dus, mar goed, jo seinen, jo man is thús, dus dy kin jo dêr miskien ek dan wol

Dus dy kin miskien ek wolris even moarns ris even komme
Ja, ja, hè, mar de sjocht der oars út as jo, no ja, trije dagen, trije, fjouwer dagen, dat jo dan wer nei hûs ta kinne. Dus.

Ja, en giet de pine dan ek? Hoe lang duorret dat foardat dat wer wat fuortgiet?

Nee, nee. Ik doar it ek net te sjen, ik hâld net fan bloed.
Nee, nee. It is ticht hear, der sit gjin bloed mear op, dus dat sil tafalle. Sjoch, en de hechtingen sitte der no noch yn en dy moatte der natuerlik nije wike ek út helle wurde. Mar goed, dat soe eventueel thús ek noch wol kinne, dus dat makket net safolle út.

No, dan komt de thússoarch langs en dy hellet dan dy hechtingen der wol út, ja.

Ja, ja, it kloppet ek wat. As ik, it kloppet wat en ja, it docht echt wol sear.

Ja, ja, ik ha sa'n ding sjoen yn plastic.
No ja, dan ha jo ek sjoen dat dat grut is, hè.

Dus it is ek bêst in grutte operaasje west. Hè, dus jo moatten et ûnderskatte dat, no, dat je dêr bêst wol even lêst fan ha. Hè, it is net sa dat je sizze no, in snee yn 'e finger en it is wer oer. Dit is echt in grutte snee, in swiere operaasje west, jo binne hielendal ûnder narkoaze west en dêr moat it lichem even wer fan werstelle.

En straks komt de fysioterapeut, dy komt hjoed noch del en dy sil mei jo sjen fan no, hoe giet it? Want jo kinne him wol drekt wer belêste, hè, sa stevich sit it wol.
Ik mei der gewoan wer op stean?
Jo kinne der wol wer op stean, dus dat is gjin probleem.

Allinnich dat hinget in bytsje fan ôf, ja, hoe't dat giet. En afhankelijk fan watfoar pine jo erfare as jo derop stean. Hè, it kin ek wêze dat it allinnich pine is omdat dy spieren even wat, hè, oan 'e kant drukt binne of der wat út rekke binne, dat de pezen even wat kwetst binne. Ja, dat is spierpine en dat is wat oars dan dat dy heup bijvoorbeeld net goed sit. Dus uh, we kinne straks even nei de wond sjen, dus dat is prima. Uh, jo seinen, jo kinne eventueel thús wol beneden sliepe. Dus dat is dan ek wol goed om fêst even te witten, want dat moatte we natuerlik wol witte foardat je nei hûs ta kinne.

Ja, want binne jo noch oan it wurk? Sitte jo noch yn it arbeidsproses?
Uh, no, ik wurkje noch twa dagen yn 'e wike. Mar dat ha ik no eventsjes stilset natuerlik. Mar uh, it is wol wer de bedoeling dat ik straks wer twa dagen yn 'e wurk gean, ja.

Want hoe lang kin sa'n heup ûngefear mei, sa'n nije heup?
It sil ûngefear sa'n fyftjin, no, gemiddeld fyftjin jier. Ja.
En dan moat hy eventueel wer opnij?
Dan soe er eventueel noch in nijen, mar dat hinget der in bytsje fan ôf hoe dik it bot sis mar, hè. Jo dijbeen, hè, it grutste bot sis mar fan it bovenbeen, dêr is sis mar dy pinne yn gien, hè, jo ha him sjoen, hè, dy pinne dy sit yn dat bot.

Dus dat hinget der in bytsje fan ôf, en it hinget der ek in bytsje fan ôf, jo binne, jo binne frou, hè, en botontkalking is wat sneller sprake fan by frouwen, dus dêr soene de artsen dan ek noch even nei sjen moatte, fan hoe it is mei jo, mei de botontkalking yn jo lichem. Want dat hat wol effekt op it eventueel noch opnij pleatsen kinne fan de nije heup.
Ja, want stel no, ik bin no fivensechstich, no, it giet fyftjin jier mei, dan bin ik tachtich. No, ik hoopje noch folle âlder te wurden as tachtich. Stel dat dy net opnij kin, wat betekent dat dan?
Uh, dan uh, kinne jo noch steeds wol mobiler wêze, allinnich dan wurdt it wol wat dreger, want dan soene jo dat gewricht net mear brûke kinne. Want dat is wol wat, no ja, in bytsje. Negatyf, no, negatyf yn 'e takomst sjen. Mar dat soe wol kinne, mar wat der dan gebeurt, is dat der bindweefsel omhinne komt en dat it wat, no, stiver wurdt en jo natuerlik net alle bewegingen mear meitsje kinne, mar dat jo noch steeds wol mei in rollator dan wierskynlik rinne kinne.
Ja, en de technyk wurdt ek steeds better, hè.
Dêrom, ja. Ja, dat seit ek niks, ja.
Dus miskien ha se oer fyftjin jier wol wer wat nijs betocht.

Ja, dus it kin ek koarter.
Dat soe kinne, ja.
En kin ik dêr no noch yts oan dwaan? Dat dy nije heup sa lang mooglik meigiet?

En dan soene je sjen moatte nei watfoar kalsium sit der yn dyn fieding.

Want kalsium soarget foar botopbou. En hoe sterker jo botten binne, hoe langer se it úthâlde, hè, dus yn syn algemeenheid, dat jildt net allinnich foar jo omdat jo no in operaasje hân ha en in nije heup, mar dat jildt eigentlik foar eltsenien. En ek foar mannen, allinnich dêr jildt it wat letter foar. Ja. En dat hat mei de hormoonhuishouding te krijen. Dus dêr kin in man ek net safolle oan dwaan.
Nee, en myn oare heup? Want dêrfan hie dokter ek sein, dy moat miskien op termyn ek noch. Dat kin gewoan?

Oké, mar dan moat ik earst miskien hjir wol fan werstelle.

En ja, as no de klachten fuort binne en jo sizze no, dat oare falt noch wol ta, ja, hoe langer dat útsteld wurde kin, hoe better dat is.
Hoe better dat is, ja.
Allinnich, hè, jo binne noch jong, fivensechstich, en ja, as it jo belemmert straks yn it bewegen, of yn aktiviteiten, ja, dan is it natuerlik wol op syn plak om dan nochris wer mei de arts deroer te praten en te sjen fan uh, moat dizze no ek noch of net? En dat kin twa kin, twa keunstheupen kin prima.

Ja, binne genôch minsken dy't twa nije heupen krije, ja.
Oké, ja.
Ja. Ja, dus dat is op sich gjin probleem. En de oefeningen hiene jo ek fragen oer, begriep ik? Mar goed de fysioterapeut komt hjoed, hè, dy komt altyd de twadde dei sis mar, de dei nei de operaasje, ek om mei jo troch te praten fan welke bewegingen net handich binne en welke wol. Hè, want ik sei sakrekt al, sokken oanlûke, dat soe kinne, allinnich de knibbel moat net te folle nei de bûtenkant.

Hy moat net út de kom sjitte sis mar.

Dat kin, mar dat kin ek mei in gewoane, mei in gewoan gewricht kin dat ek hear.
Ja, ja.

Skouder út 'e kom. Ja.
Dat is itselde, hè, dan rekke dy pezen út. Omdat no alles krekt operearre is en sa eigentlik, hè, sis mar it been even wat oan lutsen ha, hè, binne dy spieren wat oprekt en dy pezen en is de kâns dat hy út 'e kom giet even wat grutter. En dêrom moatte jo in bepaalde beweging gewoan net meitsje.
Nee. En no gean wy mei de lytsbern ek noch wolris te skiën. Kin dat straks wer mei myn heup?
Ja, it soe yn prinsipe soe it kinne moatte, ja.
Oké. En hoe lang duorret it dan dat dat, want ik sjoch it no natuerlik noch net sitten.
Nee, no it is no gelokkich july, dus dat falt ek noch ta. It skiën sil noch net gebeure, hè, dus ik tink dat dat, it skiën, dat sil toch faak yn it foarjier wêze. Meastal foarjiersfakânsje, no, dan binne je hast trijekwart jier fierder. Hè, dus tsjin dy tiid moatte we mar ris even sjen.

Is wol mooglik, ja. Der sit gjin ekstra risiko
Sjoch, wat ik sakrekt sei, dy pezen en dy spieren moatte wer even, hè, sis mar yn hun oarspronklike steat komme, hè, sadat it wer in stevige kombinaasje is. Hè, want as dy spieren der noch steeds net binne, dan kin dy der sa út. Dy spieren en dy pezen hâlde him op syn plak. Hè, en dy binne no wat oprekt en dy moatte even syn krije. Ja, en frjemde bewegingen, mar dat jildt foar my en dat jildt foar jo, kin altyd in luksaasje plakfine sis mar, hè, dat dy út 'e kom giet.
Wat is dat dan? In luksaasje?

Oké, ja, ja.
Hè, dus dat dy eins út 'e kom sjit, no.
Oh nee, dat moatte we net ha, nee.
Nee, mar ek dêrfoar jildt, as jo dat hearre fan minsken mei in skouder út 'e kom, no guon dy ha noch hiel snel der wer út en deryn, no, dan binne dy pezen eins te slop. Hè, dus as je pezen moai sterk binne en dy spieren binne moai sterk, no ja, dêr soene je de fysioterapeut ris nei freegje kinne, watfoar oefeningen binne foar my dan it tûkste om te dwaan om te soargjen dat dy spieren en dy pezen sa sterk mooglik binne?
Ja, en dy fysioterapeut, dy is fan it sikehûs, hè. En dan mei ik miskien, no, ik hoopje hjoed, mar miskien moarn of oaremoarn moat ik dan ek noch nei de fysioterapeut? Of uh?

Ja, ja. Hè, dus jo binne noch jong, dus yn prinsipe, as jo in oefenskema mei krije, dan is it oan jo om te sizzen fan hâld ik dat fol? Of hè, ha ik dêr stipe by nedich? No ja, dat is tink ik even sjen fan hoe't dat sich ûntwikkelt. Ja. Ja. Hè, en medisinen. As jo nei hûs ta gean, hè, jo binne natuerlik wat minder mobyl. Dus dat hâldt yn dat jo wol bloedverdunners noch tatsjinne krije, dus dat spuitsje we, miskien ha jo, nee, ha we hjoed noch net hân, mar jo krije hjir yn it sikehûs elke dei in spuitsje sis mar, yn 'e búk, om te soargjen dat it bloed net dik wurdt sis mar. Hè, dat.
Is dat tsjin tromboaze ofsa?
Tsjin tromboaze, kloppet, ja. Hè, en hoe mear je straks wer mobyl binne, dan kin dat ek stopt wurde. No, en dêrfoar moatte we ek even sjen oft, hè, oft jo dat sels dwaan kinne bijvoorbeeld, hè, want stel, jo gean moarn, oaremoarn nei hûs ta, dan krije jo noch in pear spuitsjes mei. Uh, en dan is it afhankelijk fan hoe snel jo wer aktyf binne.
No, ik bin sels net sa'n held.
Nee. No ja, dat moatte we sjen.
Mar dan kin miskien wol even helpe.
Ja, it binne kant en klare spuitsjes. En mar goed, dêr kinne we altyd even nei sjen as jo fan 'e middei foar de earste kear krije. Mar dat is om komplikaasjes te foarkommen, dat jo gjin tromboaze ûntwikkelje.
Nee. Nee, we moatte gjin ûngelokken ha.
Nee, seker net, nee.

Ja. Hè, en der wie ek in fraach oer dy medisinen. No ja, fierder ha jo dan gjin medisinen nedich. Hè, mar dy fraxiparine.

Ik mei gewoan wol thús ek parasetamol wol slikke?

En as ik no toch yts mei dy wond ik bin thús, wa moat ik dan belje?
Yn earste ynstânsje belje jo dan even nei de poly ta.

Dus as jo even op de linkerside draaie wolle?
Ja, doch ik. Oh, docht sear.
Ja, ja, dat is allegear stiif. Dan helje ik it verband der even ôf. En dan helje ik dat der no even ôf, ik sil it foarsichtich dwaan.
Wol foarsichtich hear, want as it fêstplakt is, dan oh.
Ja, nee. It falt ta leau ik, hè, ik ha him der al ôf.
Ja, oh ja, oh no, gelokkich, dat falt mei.

Ja, sit der gjin etter ofsa?
Nee, nee. It liket net. Hy sit hiel moai sluten, der binne allegear moaie hechtingen, dy sjogge der goed út. In bytsje read, mar dat kloppet wol, want de hûs is oan it herstellen, dus dat sil even wat tiid nimme. Ik sjoch net dat der focht útkomt. Jo ha noch in drain deryn, ik wit net oft jo dat wisten?
En hoe grut is de wond dan?

Oh, echt? Sa grut?

No, jo ha de proteze sjoen, hè, dy moat dêryn.
En watfoar hechtingen sitte der dan yn?
Uh, der sitte kramkes yn.

Dus as ik troch de dûane gean, dat giet it piipjen?
Ja, mar dan binne se der al út hear.

Ja. Mar de wond sjocht der fierder goed út, dus de pine dy't jo fiele, sil wierskynlik wêze omdat it in wond is, hè, omdat it eins de hûd stikken makke is. En it sil wierskynlik ek dy spierpine wêze, want it sjocht der keurich út, dus.
En is it ek blau?
Nee, it is noch net blau, nee. It is in bytsje read, mar dat past ek by in wond.

En moarntemoarn komt de sealarts wer en dy sil ongetwijfeld ek wer even nei de wond sjen en dan ha we fan 'e middei de drain derút helle dus dan, no ja, wurdt it ek wat makliker om te bewegen.

No, tankewol.
Ja. En hoe is it mei de toiletgong ensa? Want jo kinne natuerlik no noch net nei it toilet ta.
Nee, no, dat is in hiele befalling, soe ik sizze.

Mar it lukt op sich wol.

Ja, pisjen giet goed en ik ha noch net poept, mar it pisjen giet goed.
Bêst, ja. No ja, en as de fysioterapeut straks west is, kinne we even sjen fan hè, op watfoar termyn jo ek even nei it toilet gean kinne bijvoorbeeld.

En dan giet er wond net iepen as ik dat doch?
Nee, nee. Dy wond dy bliuwt keurich ticht, ja, nee.
Oh gelokkich. Ja, dat fyn ik altyd in bytsje spannend.

Uh, no, nee, eigentlik net.
Nee, dus eigentlik, it sjocht der goed út. De fysioterapeut komt hjoed noch langs, ik sil even in gearfetting jaan. De fysioterapeut komt fan 'e middei noch langs, we helje fan 'e middei dy drain der noch út, uh, de wond sjocht der goed út, dus dat giet moai. We ha it hân oer eventueel nei hûs ta, hè, hoe't dat der útsjocht.
Ja. En wa bepaalt dat?
Uh, de sealarts.

Ja, dus dy komt moarntemoarn wer del. No, dy kinne jo altyd even freegje, hè, wat it is. Mar litte we sizze dat der sa'n fjouwer dagen foar steane, no, dan kinne jo dêrop rekkenje. Dus dan soene jo krekt foar it wykein noch wer nei hûs ta kinne.
No, dat soe moai wêze.
Ja. En jo ha stipe thús, seinen jo al, hè, jo man. En uh, no, jo man sil yn it wykein miskien frij wêze fan it wurk, dus dat soe ek moai útkomme. Jo dochter is ferpleechkundige, dus dat helpt. Fysioterapeut jout jo oefeningen mei. Uh, der binne in oantal bewegingen dy't jo net meitsje moatte, dus dêr moatte jo noch even goed om tinke. No, en dat is it dan tink ik wol.
Ja, ja, en ik mei gewoan parasetamol slikke.
Ja, parasetamol. Dat sil de sealarts moarn ek noch wol mei jo beprate. Twa parasetamol per kear, seis oeren dertusken ûngefear.

Ja, en jo soene noch even sjen foar dy, foar dy mislikheid.
Ja, ja. Dat sil ik straks drekt freegje, want oars dan, dat duorret, om it ôf te wachtsjen tot moarn is in bytsje flau, hè.
Ja, dan bin ik hjir oan it spuien. Oh, it fielt no al sa Helemaal niks.
Nee, no, dêr binne setpillen foar, dus uh.

Ja, no ja. Dat moat dan mar.

Ja? Graach dien.